Wat bringt jo hjir hjoed?
Ja, no. Ik hie no, hè, ik sit op follybal en uh, no, dat doch ik al hiel lang. Mar ik ha no al in pear kear al de skouder út 'e kom hân. En uh, no krekt wer. en. En uh, no, it is wol slim, mar ynmiddels bin ik der hast oan wend. It is wol trije, fjouwer kear gebeurd. En de lêste kear, no, ha se him wer uh, hè, de teamgenoaten, dy ha my holpen en dy ha him der. No, dat docht hartstikke sear natuerlik. It is wol wer lukt, mar ik tink ja, in kear kin noch, hè? Mei, bist natuerlik in rare beweging oan it meitsjen mei dat follybal en alle kanten op, mar ja, uh, dit liket my toch net goed. En it is, it is echt freeslik.

Ja, juster wie it wer. En tink, no, no kin it net langer.
Nee, en hoe is it no mei de pine?
Ja, dat giet dan eigentlik fuortendalik wol in stik better, mar ja, it is echt fan ja, dy beweging bliuwt muoilik en uh, ja, ik ha it idee dat it ek wol wer der sa út kin. Mar ja, dat is, ik wit net oft ik dat yn 'e holle ha of dat it echt sa is.
En ha jo yn it ferline alris by de fysioterapeut west foar de klachten? Om te sjen oft dy spieren om it skouder hinne ek wat sterker wurde kinne?

Hè, mar ja, goed. Dy krije natuerlik wol iedere kear in opdonder as it, hè, út 'e kom giet. Dus ja, der komt telkens mear romte op.
Oh sa, ja, ik tocht fan gewoan, gewoan rêst nimme. Gewoan rêstich oan en no ja, dan gean ik wer in pear wike net follybaljen en net te bot tille ensa. Ik tink fan ja, moatte je gewoan rêstich oan dwaan.
Ja, dat is ek seker yn 'e earste wiken, hè, is dat ek wol it belangrykste, hè, jo kinne uh, brûke jo, ha jo de foarrige kearen ek jo earm yn in sling hân? Of yn in mitella?
Ja, ik hie sa'n mitella by de Kruidvat helle inderdaad.
Ja, ja. No ja, it is tink ik wol, we binne noait, we ha eigentlik altyd it leafst dat minsken metien in sling brûke, hè, dat is wat in smellere.
Oh. Oh, dat ken ik net.

Mar dat hat wat in oar effekt dan?
Ja, want mei in mitella, dan by in mitella hat eigentlik de hiele ûnderearm rêst.

Hè, en dat hoecht eins net.
Oh, sa. Dat hat wat mear.

Kin ik noch wat mear.

Hè, yn prinsipe is it wol sa dat jo dy spierbelesting tot trije maand nei de tiid fermijde moatte.
Trije maanden? Oh, dat is wol hiel lang. Ik mei sa graach follybalje.
Ja, jo binne de foarrige kearen, hoe gau binne jo wer begûn te follybaljen?
No, in wike as trije tink ik.
Ja, presys. Ja, ja. Ja, hè, ik tink wol, seker omdat it al in pear kear gebeurd is, dat it miskien wol goed is dat we even toch wol in foto meitsje litte. Om te sjen oft it kapsel noch wol yntakt is of dat der toch ynmiddels beskadigingen binne. Want dat kin natuerlik, hè, want jo sizze, it is weromset troch myn teamgenoaten. Hawwe jo teamgenoaten dêr ek ferstân fan?

Nee, presys. Mar it fielde op dat stuit wol goed.
No, net echt goed, nee. Dat die ontzettend sear, ja.
Doe't er wer te plak siet, doe wie it wer goed.
Toen wie it goed, ja.

Ja.
Tink ik. Hè, sadat we ek even in foto meitsje kinne of dat se jo my dan, hè, even in foto en dan ek even nei de ortopeed, sadat dy gewoan ek even sjen kin. Want ik kin jo no wol, hè, ik kin jo wol nei de fysioterapy stjoere, mar dy kin der ek net yn sjen.

Dus as it al beskadige is, dan moatte we miskien dêr earst even foar sjen.
Ja, ja.
Hè, dus dat we jo even trochferwize nei, nei in foto nei it sikehûs. Hè, sadat jo even mei de ortopeed toch even in plan fan oanpak meitsje kinne.

Ja. Sjoch, en as der helemaal niks oan 'e hân is en it kapsel is noch folledich yntakt en der binne gjin beskadigingen of wat dan ek mar.

Dy kinst wol traine, dy spieren?

Oh. Ah, dat wist ik, hie ik gjin idee fan, dat dat kin.

Hè, mar as der al in beskadiging is, ja, dan kin it ek sa wêze dat er beslút dat er toch earst in operaasje nedich is.
In operaasje? Oh.

Kin dat ek noch? Oh, no, dat giet net al te bêst.
Ja. Mar der wurdt earst in foto makke, earst dúdlikheid oer jaan.

Hè, en as dat net, as der niks beskadigd is, dan hoecht dat net.
Nee, no, dat hoopje ik echt net, want in operaasje oan it skouder. Brûkst him sa'n protte en alle kanten op en uh, ja, ik ha it ek wol, ek wolris hân dat dy wat stiif wie, ik tink fan no, dan kinne jo fuort net folle mear as jo dat skouder uh, net brûke kinne. Dus uh, no, dat hoopje ik dan mar net. In operaasje, jakkie.
Nee, dat hoopje wy ek net. Mar we kinne it better mar even útslute.

En dan krij ik in trochferwizing. En dan kin ik dêrmei hinne, oké, in ortopeed, ja. En dan hawwe we in foto en dan, dy, dan sjogge se oft it kapsel noch in bytsje yntakt is. Oké, no dan, ja, en as it noch in bytsje goed is, dan kin ik nei de fysioterapeut.

En oant dy tiid mar eventsjes de earm yn in sling.

En uh, toch mar rêst jaan.
Ja. No, dan sil ik sa'n sling keapje en dan uh, ik sil sjen oft ik noch in bytsje rêstich oan dwaan kin. Dat uh, no, en dan follybal.
Nee, follybalteams sil it even mei jo as coach dwaan moatte.

Sa? Sa wat?